No, goeiedei.

Ik bin foarrige wike op fakânsje west yn België en no in oantal dagen lyn, uh, bin ik miskien, ik wit it net seker, biten troch in tyk. Uh, want ik kaam derachter dat yn myn oksel in lyts brún puntsje siet mei in bytsje in reade kring deromhinne. Uh, no, bytsje sykje op ynternet, dan kaam der al gau út dat dat wolris in tikebyt wêze kin. Uh, no hat myn freondin probearre om it der mei in pinset út te heljen. Dat, dat brune puntsje sis mar. Mar uh, dat is dus net hielendal lukt, omdat in stikje deryn sitten bleaun is en in oar stik mei de pinset derút. Uh, no ha ik de ôfrûne dagen bêst wol folle spierpine spesifyk yn dy, yn. En ik ha ek koarts.
Oké. Uh, oké. No ja, want, oké, we begjinne even by it begjin. In pear dagen lyn hast him fûn, twa dagen lyn? Oké. En uh, hast ienich idee hoe lang oft er der sitten ha kin?
Nee, gjin idee, want ik wie toen ik him fûn, toen wie ik noch op fakânsje. Ik bin juster weromkaam en ik bin in wike op kuierfakânsje west, dus ergens yn dy wike hat er derop sitten, mar ja, gjin idee fierder.
Oké. En uh, hasto eigentlik yn dy hiele fakânsje yn bosken rûn, heech gers rûn?
Ja, yn in tinte slept yn 'e bosken.
Oké, dus yn, en hoe lang bist dêr west dan?

Oké, ja. Ja, oké. Uh, ja, dan is it yn dit gefal wol handich datsto in gewoane langere kuer krijst omdat we net witte hoe lang oft er sitten hat. Uh, yn ieder gefal langer dan fjouwerentweintich oeren. Uh, mar miskien ek wol langer dan twaënsantich oeren sels. Hy wie net hiel bot opblaasd, as in knikker?
Nee, it wie net in hiele dúdlik grutte tyk.
Nee, dan pleit it derfoar dat it ja, hè, ja, dat it der net hiel lang sitten hat. Yn ieder gefal net de folle wike, want dan soest ferwachtsje dat er mear, hè, folsûge wie. Allinnich ja, do witst natuerlik net presys hoe lang oft er der sitten hat.

Uh, dus dan krijst gewoan in kuer foar ja, wat is it, tsien dagen. Ek omdatst klachten no hast. Sjoch, yn prinsipe is it sa, asto in tyk hast dy't fjouwerentweintich oeren, binnen fjouwerentweintich oeren ferwidere wurdt, hast gjin risiko op besmetting, want we ha it natuerlik oer de sykte fan Lyme, hè, it risiko, hè, fan dy baktearje fan de sykte fan Lyme. Dy kin ferfelende klachten jaan natuerlik úteinlik en dat wolst foarkomme, mar ast him binnen fjouwerentweintich oeren derút helle hast, is dy kâns eigentlik te ferwaarloazjen, dus dan dogge se eigentlik niks. Uh, stel, hy hat der langer sitten, uh, mar hast him wol frij snel ferwidere, dus hy hat bijvoorbeeld yts fan twa dagen langer sitten. Uh, en hast fierder gjin klachten, hast him gewoan ferwidere. Ja, dan is it yn prinsipe, krijst in keuze. Of do kinst in profylaxe nimme, dat is dan eenmalig twa tabletten antybioatikum, of do kinst gewoan ôfwachtsje en dat plak gewoan echt, no, de kommende maanden goed yn 'e gaten hâlde en eigentlik dyn hiele lichem goed yn 'e gaten hâlde, want de sykte fan Lyme, dy kin nei in tiid, nei in pear maand sels noch in reade flek jaan of in kring dy't sich útbreidt. Moat, it is wol yts wat in reade, in grut read plak dat steeds grutter wurdt sis mar. En dat is eigentlik it typearjende foar de sykte fan lyme, hè, tekenen fan sykte fan lyme.
En fierder ek symptoamen dêrfan?
Ja, no, eigentlik is it, hè, ast inderdaad besmet wurdst, dan hast kâns op datst, no, binnen in pear dagen tot in wike inderdaad klachten krije kinst. No, yn it begjin kin dat dan wêze pineholle, koarts, pynlike spieren. En úteinlik kinst dan echt gewrichtsklachten krije bijvoorbeeld. Uh, no, op lange termyn kin it sels neurologyske klachten jaan, hè, dat bijvoorbeeld it sicht ek feroaret. Mar dat is faak, hè, op lange termyn dat it dy klachten jaan kin. Kin, mear op neurologysk gebiet. dus. Dus op sich, uh, ja, ast in tyk langer hân hast en do hast no ek klachten, is it toch wol saak om derfoar te soargjen datsto in langere kuer krijst, dus eigentlik út te gean fan in besmetting op dit momint.

No, dan krijst in kuer foar tsien dagen, dy moatst inderdaad tsien dagen achter elkoar nimme, dat is dan wol belangryk om dy echt op te meitsjen, op te meitsjen ek. En ja, dat is eigentlik om te soargjen dat dy baktearje dy'tsto by dy hast deagiet.

No, yn prinsipe gean se derfan út dat dy kuer afdoende wêze moat.

Hè, datst it dêrmei fuortkrije kinst. Kinst. dus dat is de bedoeling. Dus ja, do hast it no natuerlik, bist der frij snel toch noch by, hè, dus dan beslute we no al tot dy kuer. Stel, hy soe der koarter yn sitten ha, do witst fan hé, hy hat der twa dagen yn sitten, mar hy is wol wat read deromhinne, want as in tyk sich fêstbyt, dan spuitet er earst wat speeksel yn, krekt as mei in mich bijvoorbeeld, ast in miggebulte hast, dêr krijst wat jokte fan. Hè, dat is in soad bloedfertinner sis mar, dat er makliker it bloed opdrinke kin, mar dat wol niks sizze oer in besmetting mei Lyme. Hè, dat is altyd frij normaal, hè, dat der in read bultsje komt. Mar dy readheid moat sich net útbreide.
Ja, der sit no wol in lytse kring omhinne.

En dy kop, dy sit der ek noch yn.
Ja, dy kop, dat gebeurt wolris faker, it is bêst wol lêstich om in tyk helemaal goed te ferwiderjen ast der net in júste pinset foar hast bijvoorbeeld. Uh, dat kopke, dat kin deryn sitten bliuwe, dêr soe ik my gjin soargen oer meitsje. Dat is krekt in bytsje as mei in splinter, it lichem wurket dat fansels wol út, it besmettingsgefaar is dan wol gewoan foarby. Dus dat hat gjin ekstra besmettingsgefaar dêrfan. It is allinnich sa, ast der sels hiel bot yn peuterjen giest, ja, dan hast in protte weefselskea op dat plak en dan hast júst wer mear kâns op ynfeksje fan oare baktearjen fan, fan. Hè, dus wy advisearje net om dêr noch hiel bot yn te peuterjen, om dy kop derút te krijen.
Uh, no, moat ik fierder dan no dan ek noch, noch wat dwaan? Behalve dy kuer even yn 'e gaten hâlde, is der yts dat ik dwaan kin om it miskien better te meitsjen?
No, yn prinsipe is it belangrykste om gewoan dy kuer te nimmen en miskien foar de takomst, ja, is it hiel goed om ast dan yn 'e bosk of yn it hege gers kuierjen giest, om toch, ja, mei klean, hè, gewoan in lange broek, lange mouwen, de broek by de sokken yn of by de learzens yn, hè, datst minder gau besmetting krijst. En dan elke dei toch goed dyn hiele lichem neisjen. Hè, in tyk dy kin sich yn prinsipe oeral fêstbite, mar se ha wol foarkar foar ploaikes. Hè, dus achter de earen, yn 'e ljisken, yn 'e oksels, yn 'e hoksen, hè, dat soart plakken, dêr, dat ha se it leafst eigentlik. Dus kontrolearje dy elke dei dan goed op tiken en dan, ast wol ien fynst, dan sa gau mooglik ferwiderje. Hè, dat is ek om te foarkommen dat sa'n tyk langer sitten bliuwt. Hè, datst him binnen fjouwerentweintich oeren ferwiderje kinst, ja.
Ik ha wol mei DEET brûkt, ynsektespray sis mar, dat ha ik de hiele wike wol brûkt eigentlik.

Uh, ja, it feit dat ik dus koarts en spierpine ha, dat is net, is dat normaal by in tikebyt? As it der al langer sit?
No ja, dat, dat kin dus duide op in besmetting mei sykte fan Lyme.
Ja, en as it dat net wêze soe, soe dat dan noch steeds sa wêze, of?
Hoe bedoelst?
No, stel, it is net de sykte fan Lyme, soe ik dan noch steeds koarts ha en pineholle?
Dy fraach, dy snap ik net hielendal.
As ik, as it, want it hoecht natuerlik net sykte fan Lyme te wêzen.
Nee, it kin ek tafal wêze.

Datst yts oars yn 'e leden hast. Mar ja, dat, dat pakt dyn lichem dan fansels wol. Hè, en do krijst no ek in kuer omdat it wol miskien sykte fan Lyme wêze kin. Hè, omd dat toch út te sluten, hè, datst dêr op lange termyn klachten fan hâldst, krijst no dy kuer yn ieder gefal wol. Uh, ja, as de klachten komme fan in firus, sil dy kuer helemaal niks dwaan. Want in firus, dêr kinst mei antybioatikum niks oan dwaan, hè, dat docht niks, dat moat it lichem echt sels oerwinne. Ja, stel, it soe in oare baktearje wêze, dan hast ek wol grutte kâns dat de antybioatikumkuer ek dêr wol wat tsjin docht.

Ja, lûk dan mar oan 'e bel, ja. Dan moatst mar even wer belje, mar ik ferwachtsje eigentlik dat it wol gewoan, hè, gewoan oergiet, ja. Ja. En hâld dan ek gewoan de kommende tiid dyn hiele lichem yn 'e gaten, hè, net allinnich it plak wêr't de tyk biten hat, mar hiel seldsum, mar it komt wolris foar dat in plak, in reade ring op in oar plak op it lichem komt. Dus net allinnich op it plak, hè, kin it op it plak wêr't de tyk biten hat, mar it kin ek ergens oars ûntstean. Dus moatst eigentlik dyn hiele lichem it kommende healjier dan yn 'e gaten hâlde. Minsken freegje ek wolris om bloedûndersyk. Dat dogge se eigentlik noait, omdat it hiel weinich útslute kin, want it is lang net altyd oan te toanen yn it bloed, dus stel, do soest bloedprikke en it bloed seit fan der sit gjin besmetting, dan wol dat noch net sizze dat der echt gjin besmetting sit.

En stel, do soest bloedprikke en der komt wol in besmetting út, bijvoorbeeld nei, hè, fiif maanden ofsa, uh, ja, dan, en der komt wol wat út, dat wol dan net sizze dat it oer dizze besmetting giet, dan koe dat miskien ek noch wolris in âlde besmetting wêze. Want dat.
Ja, dus dat seit niks, eigentlik.

Oké. No, dan hoecht dat yn elts gefal net. Dan, no, dan sil ik it fan no ôf mar even oansjen. Dankjewol.